No oan. No, goeiemiddei, wolkom. Uh, jo binne trochferwiisd troch de húsarts, uh, mei klachten oer, oer eangst. Soene jo dêr wat oer fertelle kinne?
Ja, uh, ja ik snap der eigentlik neat fan, want ik, ik koe altyd alles dwaan en ik moat sizze, ik kom eigentlik net mear bûten de doar.
Nee.
Ik gie froeger gewoan op stap, mocht graach winkelje, gie allinnich op fakânsje, ik wie in hiel aktyf persoan. En oardel jier lyn, toen ha ik wol in burn-out, want ik wurke yn 'e berne-opfang, en der wiene eigentlik te weinich minsken tink ik. Ik wit dat ik wol in bytsje in perfeksjonist bin, ik wol it hiel goed dwaan en der wie eigentlik foar myn gefoel gjin tiid ynromme foar de bern.
Nee.
Dat duorre my, of it boude steeds mear op en toen bin ik ûnderút gien en eigentlik tsjin dy tiid bin ik net mear oan it wurk west. Uh, mei as gefolch, it fljocht my allegear oer. Sadree't ik dêr, en it is op ien of oare manier, is it steeds erger wurden. Uh, mar as ik no deroan tink dat ik straks wer hjir de doar út moat nei hûs ta en ik moat nei, nei, hè, ik ha in freondin frege om my, hè, dy stiet foar my klear, mar.
Ja. Mar it moat net sa wêze dat dy alle kearen jo begeliedt fan doar ta doar.
Nee, nee. En it har freegjen is ek al in grutte, grutte stap foar my.
Ja, dat snap ik.
Uh, mar uh, it is begûn, ik wie in kear oan it winkeljen en yn ien kear krige ik hertkloppingen. En ik moat, no ja, it swit bruts my út, uh, it fleach my allegear oan en toen bin ik ek noch flaufallen en dat, ik fûn it ferskriklik. En toen wiene der, toen wie der allegear gedoch om my hinne, want ja, ientsje hie ien-ien-twa belle en noh, en achterôf wie it niks. Mar ja, elke kear as ik no nei bûten ta gean, dan merk ik fan no, dit moat my net wer gebeure. En sa ist eigentlik steeds in bytsje, bytsje erger wurden en ja, wat ik sis, mei hertkloppingen en mei as gefolch dat ik eigentlik allinnich mar thús sit.
Ja. En wat, wat fiele jo dêrby?
Uh, no ja, emosjoneel makket my dat wol hiel verdrietig, hè, it fielt oft dat ik net mear deselde bin as dy't ik wie.

Op in gegeven momint kamen se wol en ja, miskien dat dy ek wat te drok mei hunsels, mar it makket je, it makket je iensum.
Ja. Ha jo it idee dat jo it ferhaal kwyt kinne by jo freonen of famylje?
Noh, by myn, by myn heit en mem net echt, want dy binne, dy binne sa besoarge oer alles, dus as dy ek mar in bytsje it idee ha dat it net goed mei my giet, dan uh, nee, dat fielt net helemaal. Nee. En ik ha ek noch in broer, dêr kin ik, ja, dy wol wol nei my lústerje, mar dy is sa praktysk. Hè, dan seit er, kom op Femke, do moatst gewoan, do moatst de doar út. Hè, gewoan dwaan. Net betinke dat it, hè, dat wie toen. Ast aanst itselde tinke giest, dan wurdt it in self-fulfilling prophecy, hè, dat soart. Mar je kinne der niks mei. Dat, dat, dat helpt my net.
Hy begrypt jo net.
Nee. Nee, hy snapt net wat, dat it echt wol hiel erch eangstich is en dat je it idee ha dat je deagean. En dan kin ik wol tsjin mysels sizze, dat is net sa, mar sa fielt it net.
Nee. En wêr binne jo eangstich foar?
Ja, dat wit ik eigentlik net. Dat fyn ik sa frjemd. It is, uh, ik tocht altyd dat ik net bang wie foar minsken, mar uh, ik tink wol dat ik bang, ja, foar minsken op sich net, mar drokke, ja, as ik ergens frjemd bin. Ik sit op in, ja, der binne allegear oare minsken om my hinne, dy't ik net kin.

Ja, dat fyn ik wol in lêstige fraach. Ik merk wol, it fielt asof ik in bytsje bûten alles stean. Froeger die ik mei, fûnen se my gesellich, en ik ha it idee dat ik der net helemaal mear ta doch. Dat ik net mear helemaal meidoch? Dat ik der net mear ta doch. En uh, ja, wat sil ik sizze, ik merk ek wol dat freondinnen, ja, ik doar ek net mear mei, hè. Dus dan yn it begjin noch in gesellich groepke, en no dogge we ús dingen en ik merk ek wol dat se my soms net iens mear freegje.
Nee. Dat je eigentlik in bytsje bûtensletten wurde.
Ja. Ja. En oan 'e oare kant, as ik gewoan rasjoneel neitink, dan tink ik, no Femke, ja, dat is ek net sa frjemd, want do seist altyd nee. Hè, en do doarst ek net. Dus ja, wêrom soenen se dy noch freegje?
Ha jo it gefoel dat jo josels in bytsje rjochting in isolemint wurke hawwe?
De iene kant fan my seit fan wol en de oare kant dy seit fan hé, fan wêrom binne se der net foar my? Hè, dus dat, ja.
Ja, ja. Dat begryp ik. Wienen se der wol foar jo yn 'e tiid fan 'e burn-out?

Dat is, uh, it is miskien ek wol, ja, ik wit it soms ek net. Miskien, miskien fine se my ek wol net mear gesellich. Ik bin miskien ek net mear gesellich.
Nee. Hawwe jo, tinke jo, sels ynteresse yn gefoel en it libben fan jo freonen op it momint? Stelle jo dêr sels ek fragen oer? Nûgje jo hun, nimme jo sels ek inisjatyf dêryn?
Ik tink dat dat, uh, seker yn it begjin fan 'e burn-out, toen hie ik net sa hiel folle behoefte om ergens nei te freegjen.

Net yn in posysje om dat te dwaan, sis mar.
Nee, toen hie ik net de romte om ek noch oer in oar nei te tinken.
Nee, dat snap ik.
Dat wie gewoan even, ik hie al genôch oan de dei sels. Hè, it fan bêd kommen, dat wie wol in, in aktiviteit op sich.

Dus dat uh. Nee.
En hoe sjocht jo dei, ja, jo deistich bestean der no út? Kinne jo foar my in standert dei sketse, wat der dan allegear bart?
Ja, alle dagen binne itselde. It is, ik, uh, ik probearje op te stean, no ja, in bytsje op tiid op te stean, healwei njoggenen. Mar dat fyn ik bêst wol lêstich. Ja, as ik it echt eefkes net sitten sjoch, dan is it ek wolris tsien oere, of tsien oere is dan ek noch op tiid, mar dan is it tsjin tolven. Mar ik probearje dat wol. No, ik ha leaf, lyts túntsje. No, dat fyn ik wol hiel fijn om dêr wat, wat mei beuzich.

Ja. En ik mei graach puzelje, woordzoekers en dat uh. Ik ha al hiel wat woordzoekers, ha ik oplost. En uh, no, itensieden fyn ik ek altyd noch wol, wol leuk. Mar it jout ek wol wer stress, want moatte je dan, no ja, ja, itensiede en boadskippen dat, ja, op in frjemde manier ha ik dat ek linkt. Dus ja. As ik dan krekt net dat yn 'e hûs ha wat ik, wat ik ha moat.
Ja, hoe dogge jo de boadskippen? Dogge jo dat sels, of?
Uh, thuisbezorgd.

Foar de doar ôflevere.

Dat is altyd deselde?
Faak wol, ja.

Ja, ja. Dat, en dat mis ik, dat mis ik ek.
Ja. Uh, wat is foar jo de grutste stap as jo neitinke oer nei bûten ta gean?
Ik, ik wurd ek al in bytsje bang foar wat der gebeuren giet. Hè, omdat ik steeds dy eangstoanfallen ha, bin ik fan te foarren al bang dat it my wer gebeuren giet.

En ik wit ek net wat ik der tsjin dwaan kin. Dus ik, ik ha wol echt it idee dat ik no yn in sirkeltsje sit wêr't ik sels yn ieder gefal net mear út kom.
Nee, en dêrom binne jo hjirre.

Wat bart der mei jo as jo uh, in panykoanfal hawwe?
Uh, it begjint mei, uh, hiele switterige hannen en ik wurd ûnrêstich fan binnen. Uh, en, en as it echt trochset, ja, dan, dan ha ik in hert, ik ha noch noait in hertoanfal hân, mar sa fielt it wol. Ik kin hiel muoilik ademhelje en it is hiel gek, mar soms is it krekt of sjoch ik net goed mear, dus dan, ja.
Dan wurdt it in bytsje swart foar de eagen.
Ja. Ja.

Ik wit it eigentlik net, hoe't ik dêrút, de kearen dat it gebeurd is, wienen der altyd minsken dy't tsjin my sizze dat ik rêstich ademje moat. En wat ek wol fijn wie, op in gegeven momint, hie ik wol in freondin, dy siet ek even tydlik sûnder wurk dus hie ek wol tiid om oeral mei my hinne te gean, en dy prate in hiel soad tsjin my, sadat ik wat minder derop gefocust wie. Ja. Dat holp altyd ek wol.
Oké. Dat der dan minsken om jo hinne stienen op it momint dat jo sa'n panykoanfal hienen, fûnen jo dat noflik? Of hiene je leaver soks fan gean mar fuort?
Unbekende minsken fûn ik hiel ferfelend.

Mar ientsje dy't bekend is en dy't ik fertrou, dan joech dat altyd wol steun. Dan wist ik wol fan goh, hé, dy, hjir kin ik op leune. Dat fûn ik dan wol in fijn gefoel. Ja, en wat ik ek hiel ferfelend fyn as ik bûten bin, hè, dat merk ik, as ik mei ientsje fuortgean en we gean nei in bosk te rinnen, dan is dat foar my oars as wannear't ik nei in stêd gean.

En wannear't ik nei de kermis gean, dan kinst my helemaal opfeegje, dat, dat hoech ik net. Dan gebeurt der safolle om my hinne en dan is it krekt of kin myn holle dat net mear folgje, wat der allegear gebeurt.
Fanwegen de drokte.
Ja, dan komt der safolle binnen en dan is it krekt of, ja, wurd ik dêr noch senuwachtiger fan en dan, ja, dan krij ik it wer benaud en ja, dan ha ik it it idee dat der wer in oanfal komt. Dan is it krekt of giet it allegear wat sneller.

As ik yn 'e bosk bin of we rinne nei it strân ta, ah, dat, dat fyn ik moai.
Ja. Mar net.

Nee, nee. Net as it tritich graad is mei de boat nei Amelân en uh.
Nee, nee, oh god, as ik it parkearterrein al sjoch, dan tink ik fan no, dat uh, nee.
Dit moat mar net.
Nee, dan rin ik al fuort. Mar by de dyk del rinne en noh, gewoan as it in bytsje moai griis waar is en noh, en lekker rêstich. Dat fyn ik wol hiel fijn, ja.
En uh, nimme jo ek medisinen?
Nee, nee. Ik ha tidens, toen yn 'e burn-out, toen ha ik wol medisinen hân, dat wie antydepressiva. Mar welke pillen it wienen, dat doar ik net mear te sizzen.
Hokker wjerslach hienen dy medisinen op jo?
No, earst fielde ik helemaal niks. Hè, de bywurkingen dy fûn ik wol heftich, dus dy makken my ek, je fielden je net mear sa djip allinnich, mar ik fielde ek net blijheid of sayts.
Gjin eufory.

En uh, en ik wie der wol mislik fan. Letter hat my dat wol holpen. It joech my wol dat setsje dat ik tink, dat ik ek wer wat dwaan koe. En dat ik wer yn beweging kaam.
En dy medisinen slikke jo no net mear, seinen jo?
Nee, dy ha we toen wer ôfboud.
Oké. En soenen jo soks wer wolle? Of tinke jo fan dat haw ik achter my litten, ik wol it eins leaver op eigen krêft dwaan no?

En de afhankelijkheid fan dy medisinen, dat, dat fyn ik wol.
Ferfelend.

Ja, dat, ja, miskien in stikje fan ja, falen? Dat je it sels net kinne?
Oké. Tinke jo, dit is miskien in bytsje in nuvere fergeliking, mar tinke jo dat as in kankerpasjint de gemoterapy wegeret, tinke jo dan ek dat dat, om deselde reden, dat er tinkt dat er it op eigen krêft kinne moat, tinke jo dan ek fan dat is logysk?
Nee, nee, helemaal net. Mar ja.
It is toch oars yn jo holle.
It is hiel oars, ja.
Ja. Op in bepaalde manier wol, mar op in oare manier is it fansels wol in steuring, it is wol in sykte. As je, it sit yn 'e holle, mar dat betsjut net dat it der net is.
Nee, mar dan freegje ik fan wat, wat, wêrtroch ha ik dit dan opiens? Ik bin achtentweintich jier, hè, ik sit no by, dat ik thússit, trije jier, mar hè, oardel jier ha ik dat hân. Mar dêrfoar hie ik in leven wêrfan ik, ik wie altyd aktyf.
Ja. Ja, in burn-out kin fansels wol in traumatyske ûnderfining wêze. En it hieltyd ôfbouwen fan sosjale kontakten kin wol liede ta isolemint en it is hiel dreech om wer op te bouwen wat earder ôfboud is.

Fan trochpakke.
Trochpakke. Ja. Dus it is, uh, it is wolris frjemd dat it, dat it no net lukt.
Nee. Soenen jo it wol, uh, soenen jo it wol akseptearje kinne dat it in langer trajekt wêze kin?

Ja. Dat is it doel. Oké.
Ja, ik wol gewoan wer meidwaan yn 'e maatskippij. Ik wol der, ik wol der wer stean.
Ja.
En ik tink wol dat ik it hiel muoilik fine sil as de stapkes sa lyts binne, dat je bijna gjin idee ha dat je foarútgean.
Nee. Mar it kin net fan hjoed op moarn.
Nee, dat, dat snap ik. Dat is.
No, jo jouwe sels ek oan, jo komme der sels eigentlik net mear út. Uh, it is in, ja, eins in soart fisieuze sirkel dêr't je yn telâne kaam binne.

No, dêr giet wol in tiid oerhinne. Mar dat giet, dat giet mei lytse stapkes. Mar eltse stap foarút is wol in stap foarút.
Ja. Ja. Ja, ik tink ek wol dat ik dat lêstich fyn. Mar ik wol wol.
Ja. Wat ha jo sels al besocht om, om wer funksjonearje te kinnen? Om wer de persoan te wurden dy't je eartiids wienen?
Uh, ja, ik ha wol, earst ha ik in hiel soad probearre om toch gewoan steeds nei bûten te gean, mar it kaam steeds wer werom. En dat makke ek wol dat ik tocht fan hé, dit wurdt him net. En toen tocht ik fan no, miskien moat ik gewoan wol gewoan rêst ha. Gewoan even alles niks. En dat is it ek net.

En dêrom sit ik eigentlik no hjir, dat ik tink fan no, de oplossingen sels ha ik net.
Nee, en dat moat hjirwei komme.

Wat úthelje.
Ja. Mar, sa'n trajekt, hoe soe dat der dan útsjen? Wêr, wêr moat ik, wêr moat ik oan tinke?
Ik tink dat it wichtich is dat we earst ta de, sjoch, dit is in ferkennend petear, dus wy meitsje no kennis mei elkoar, uh, ik lear jo kennen, ik lear jo achtergrûn. En hjoed kinne we net ta in oplossing komme, mar we kinne hjoed wol in lyts bytsje in rûte útstippelje. Dus we kinne wol sizze, no, nei hjoed planne oer in wike of oer twa wike, planne we in folgjend petear yn, en yn 'e tuskentiid kinne jo dizze en dizze stappen ûndernimme. Bygelyks, we prate bygelyks ôf dat jo ien kear yn 'e wike uh, nei de bosk ta gean om in kuier fan in oerke, of soks. Dat binne de earste lytse stapkes dy't je dwaan kinne. Uh, en as jo it dreech fine om minsken tsjin te kommen of fia drokke, ik wit net hoe't jo wenje, oft jo yn 'e buert fan 'e natuer wenje of yn 'e stêd, dat makket fansels wol ferskil.
Ja, helaas wenje ik yn in stêd. Myn dream is noch wolris om bûtenút te wenjen, mar dat sit der no net.
Op it stuit net.

Uh, want, no, as je muzyk opsette dy't je sels rêstich fine of dêr't je je noflik by fiele, kinne je je wol in bytsje ôfslute fan de bûtenwrâld.

Nee, as ik yn myn hûs bin net, nee. It is goed isolearre, rêstige buert, dat uh.
En bûtendoars? Fine jo dat ferfelend?
Uh, no ja, as it drok yn 'e stêd is, dan fyn ik dat wol ferfelend.
Uh, no goed, dêr soenen eardopkes of in sinnebril et cetera helpe om de prikkels wat dempe te kinnen. No, en dan prate we bygelyks, oer twa wike prate we wer ôf en dan kinne we dan in dúdliker trajekt eins útstippelje en tegearre útfine fan wêr wolle jo no eins nei ta? Wat kin ik foar jo betsjutte? Wat is it doel? Want lang om let, ik kin jo in trún yn 'e goede rjochting jaan, mar jo moatte it sels dwaan. Jo moatte sels de stappen ûndernimme en dêrby wol ik fansels wol helpe. Uh, en dan gean we sesje per sesje, besjogge we, ja, hoe't it ferrint, hoe't it giet.

No, ik tink dat it goed is dat we begjinne yndividueel en dat we op termyn faaks wol rjochting in groep gean kinne. Uh, dat jo ek minsken moetsje kinne dy't eins itselde trochgean, dêr mei elkoar oer prate kinne, dat binne dochs minsken dy't jo, no ja, wierskynlik goed begripe kinne en foar jo sil it ek in noflik gefoel jaan, kin ik my yntinke, dat je minsken treffe dy't itselde trochmeitsje as wat jo trochmeitsje.
Ja, dat je net altyd hoege út te lizzen wat it, wat it gefoel is.
Nee, omdat elts dy't dêr dan sit dat ken. Uh, ik tink wol dat dat faaks no noch in bytsje te betiid is, omdat jo noch oanjouwe dat jo it noch wol ferfelend fine as der ûnbekende minsken yn 'e buert binne as jo jo kwetsber fiele. Uh, dus ik tink dat we dat oer in pear sesjes wer ris beprate kinne, mar dat is grif in opsje foar uh, foar de takomst. Uh, jo seinen, jo helje noch wol wille út it túnkjen. En út itensieden en út puzeljen.

Ja, froeger mocht ik ek hiel graach drave.
Drave. Oké.
Ja. Allinnich ja, de eangst dat it tidens it draven gebeurt, dy is helaas wat te grut wurden. Mar dat fyn ik altyd wol hiel fijn, ja.
Hoe lang, hoe lang lyn binne jo foar it lêst te draven gien?
Oh, dat is ynmiddels echt wol in trije jier lyn.
Trije jier lyn. Oké. Dus dat is net, dat is wol echt fuortsakke. It sit net mear yn jo deistich patroan.
Nee, myn kondysje is echt wol, wol fuort. Mar as it my oait wer lukt om dat wer op te pakken op de iene of oare manier, ja, dat soe ik wol hiel erch fijn fine, ja.
Uh, wat dogge jo no om yn beweging te kommen?
No ja, uh, ik bin wat yn 'e tún beuzich, mar foar de rêst net in hiel soad.

Nee. Net spesifyk en dat ik sport, want ja, dan moast ik ek wer bûten de doar en ik hold helemaal net safolle fan de sportskoalle of sayts.

Nee. Fanwegen de minsken? Of?
Nee, dêrfoar, ik fûn de skoalle ja.
Ja, kin ik my yntinke.

Uh, merke jo dan ek dat jo op bêd gean en eins noch te folle, uh, enerzjy hawwe? Fysike enerzjy?
Nee, myn holle is de hiele dei eigentlik wol wurch.
Oké.

Ja. Dus de holle stiet ek net nei bewegen?
Nee, it is wat dûbeld. As ik tink oan de tiid dat ik drave koe, dan tink ik fan hearlik, en as ik no tink fan oh, ik moat dat dwaan, dan wurd ik der al wurch as ik deroan tink.
Ja, presys.
Ja, dat is it wol. Mar ik merk wol dat ik op in punt kaam bin dat ik tink fan ja, ik wol, ik wol wer werom, ik wol it paad wer weromfine.

Uh, ûnrêstich. Ja. Faak wekker.

En, en, en moarns it idee dat je de hiele nacht wekker binne en sis mar, uh, tsjin sân oere, dan falle je yn sliep en dan, uh, hè, want ik set wol altyd in wekker omdat ik tink fan no, ik moat mysels wat yn it ritme hâlde.

Jo fine it dreech om moarns út bêd te kommen?
As ik sokke slechte nachten hân ha wol, ja. Ja. Ja.

Uh, ja, uh, mar ek dêr, ik ha wol meimakke dat de afhankelijkheid fan dy slieppillen.

Dan, ja, dat helpt my ek wol wer wat sjen.

Dus ik tink dat, it is net dat ik der net foar iepenstean, mar dan wol ik wol hiel graach goed oerlizze fan hoe, wat is handich en wat is ferstannich dêryn. Want ik wol net wer dat ik helemaal net sliepe kin sûnder dat ik in pil ynnommen ha.
Binne jo ferslavingsgefoelich? Neffens jo witten?

Uh, by dy slieppillen murk ik wol dat it, afhankelijkheid wer, en dan ha ik soks fan ja, dan kin ik sûnder dit piltsje net mear sliepe, dat dat, dêr wurd ik ek wer ûnrêstich fan.
Ja. Eins wie it, komme je wer yn in sirkel telâne.

Nee. En jo roke net seinen je?

Drinke jo wolris alkohol?

Ja. En no, jo binne no al even net mear op in feestje west? Nee. En uh, drugsgebrûk?
Nee, nee dat, sjoch, ik fyn it wol wat eng om de kontrôle te ferliezen, dus. En mei drugs ha ik altyd sayts fan no ja.

Nee, dat fyn ik wol in bytsje eng.
Oké.

No, dat is in goede saak, soe ik sizze. Dat moatte we moai sa hâlde. Uh, en wat iten en drinken oanbelanget, wat ite en, wat ite en drinke jo gewoanwei op in dei?
Ja, moarns mei ik graach Brinta ha. En uh ja, middeis in pear stikjes bôle.
Oké. Ja.
En griente út eigen tún.

Ja, griente út eigen tún.

Oké. En jo hâlde fan itensieden seinen je.

Ik fyn it hiel leuk om bôle te bakken.
Bôle te bakken.

Oké, en dan gean je hielendal sels uh.
Hielendal sels bakke, ja. Dan rûkt it lekker.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

Dat jout jo wol in bytsje in gelokje, in geloksmomint.
Ja, ja. Dat is wol wat ik leuk fyn, ja.
Oké. Uh. Hoe, hoe sit it mei, mei jo partner? Hawwe jo in partner?

Ha jo dy hân?

Nee. Dus ek net yn 'e tiid fan de burn-out.
Nee, nee, nee.
Uh. Is dat eat dat je wolle? Of fine je it wol noflik om allinnich te wêzen?

Mar ik besef my ek wol dat ik op dit momint net echt in ynteressante partner bin. Dus ja.
Dus dat is no noch in stap te fier, mar dat soe in moai doel wêze.
Ja, ja. Bringt my wol op de fraach, want ja, ik bedoel, as it my jûn is, soe ik hiel graach mem wurde wolle. Mar binne eangsten, of panykoanfallen, is dat yts, is dat chronisch? Hè, lêst fan hawwe? Want ja, as ik letter mem bin mei allinnich wat panykoanfallen, dat liket my ek net fijn. As ik bern ha, is it erflik?
Uh. It kin wêze dat minsken dy't lêst hawwe fan eangststeuringen of oare, ja, oare klachten dy't ek ferbân hâlde mei depresje, dat dy erflik binne. Komt it by jo yn 'e famylje foar? Ha jo âlden, pakes en beppes hjir ek lêst fan hân?
Nee, wat ik, hè, wat ik sei, myn heit en mem, dy binne altyd, meitsje wol hiel erch besoarge.
Ja. Oké. Mar dy ha sels nea in burn-out hân of depressive klachten?

Nee, oké.
Ik praat ek net in hiel soad yn 'e famylje.
Net oer gefoel?

Ja, it soe kinne dat it, uh, dat it erflik is, mar dat is lang net sa yn alle gefallen. Uh, der wurdt in soad ûndersyk nei dien mar it is wol, der komme ferskate útkomsten út, dus it der is noch net ien line yn te lûken. Dus se kinne net sizze, noch, fan ik haw in, jo hawwe in eangststeuring, dat krijt jo bern ek. Of jo hawwe in eangststeuring, dat krijt jo bern net. Dat is net mei wissichheid te sizzen. Der bestiet in kâns, mar der bestiet likegoed in kâns dat it net sa is. Dus as jo hiel bot in bernewinsk hawwe dan soe ik op persoanlike titel sizze, dêr hoege je it net om te litten. Uh, en in eangststeuring hoecht ek net, hoecht absolút net groanysk te wêzen, jo komme hjir no, jo sette de earste stap, uh, mei elkoar sykje we nei in oplossing ta en dan wurkje we moarn nei betterskip ta. Uh, en dan gean we mei elkoar ek wurkjen oan in, ja, om in duorjende, om in duorjend betterskip, dat jo op termyn hjir net wer lêst fan krije. Dat jo betiid de klachten herkenne, stel it soe wer barre, hè, wolle jo, wolle jo lang om let wer oan it wurk?
Ja, hiel graach. Ja, dat jout toch wol it gefoel dat je meidogge yn de maatskippij. En ik ha no sa erch it idee dat ik stean. En ik bin ek net sa, ik bin ek net opfoed om niks te dwaan. Dus it, it is, it is, ik wit wol dat myn heit en mem, hè, dat myn âlden it begripe, dat ik, dat it net kin. Mar ik wit ek dat se sayts ha fan hé, uh, hè, je hearre te werken. Ik bin achtentweintich, ik bin hartstikke jong.

Ja, dan hearre je net, net sa lang thús te sitten.

Oké.
Ja, dat jout my wol in hiel soad foldwaning. Mar ik wol net wer wurkje op in plakje wêrby't ik it idee ha dat ik net dat dwaan kin hoe't ik fyn dat it soe moatte.

En ik ha it noait erch fûn om it drok te hawwen, mar dat je, no ja, dat je net iens mear tiid ha om de luiers op tiid te ferskjinjen en dat je sjogge dat in berntsje wat ekstra oandacht It kin gewoan net, omdat je safolle op 'e, op 'e groep ha. Nee, dat wol ik net wer. En ik fyn it wol hiel muoilik om myn grinzen oan te jaan, hè, dus, ik wie altyd wol degene wêrfan't se seinen, goh Femke, kinsto noch in ekstra tsjinst draaie? Of kinst noch in bytsje langer bliuwe? Kinst in bytsje earder komme? Want it, it fielt sa, ja, dy bern dy binne afhankelijk, hè, dy ha in afhankelijkheidsrelatie.

Sjoch, as ik yn 'e bakkerij stean, net dat ik yn 'e bakkerij stean wol, mar as ik yn 'e bakkerij stean en ja, dan wurde de bôlen net bakt, mar it is gjin. Sneu foar de minsken, mar dan moatte se mar ergens oars hinne gean.
Ja, dy kinne earne oars wol bôle krije. Ja, eksakt.

En in baby, dy krijt net fan in oar in skjinne luier.

Nee, eksakt.

En dan ha je boaze âlden, dat ha we ek hân. Dan, ja, dan, dan, wie it belied om wat earder bern nei hûs ta te stjoeren dy't siik wienen boaze âlders, want ja, dy hun dei seach der opiens ek oars út. Dat soart dingen fûn ik wol hiel lêstich.
Hienen jo it idee, hoe grut wie it dêr't jo yn wurken by de berne-opfang?
No, wy stiene eins, offisjeel soenen we mei fiif liedsters sis mar op twa groepen stean moatte. Mar yn 'e praktyk stiene we der ek wolris mei syn twaën.

Mar ha jo it idee dat dy organisaasje der ek, uh, no ja, ferantwurdlik foar wie dat jo yn in burn-out telâne kaam binne?
Ja, ik tink wol dat sy yts op myn skouders setten dat eigentlik net, net oké wie.
Nee. Ha jo dat tidich oanjûn? Of realisearren jo je dat eins pas te let?
Ik ha altyd wol sein fan jonges, dit kin net, dit moat oars. En ek wol sein dat ik it swier fûn. Dat it net mear lukte en dat it ek net oké wie dat bern dan mei in fize luier nei hûs ta giene, en dat dan ek de âlders wer boas. Hè, dus je ha sels al it gefoel fan no, it lukt my net, mar je krije ek noch it kommintaar fan de âlders fan hé, ik betelje jim en myn bern dy hat in brune kont fan hjir tot Tokyo.

Nee, dan jout it wol it gefoel dat je oeral tekoartsjitte sûnder dat je, ik kin it ek net helpe dat we der mar mei syn twaën stean. En uh, ik hie ien kollega trije ja, dy wie wol maklik, miskien ek wol goed foar harsels, dy sei gewoan fan ja, mar ik ha de fakânsje pland. Dat dy no net komt, dat is net myn ding.
Nee.
En ik wie de iene, ja, ek mar it bedriuw ek wol in hiel grut gebrek. Dus ik fielde my altyd ek wol hiel loyaal nei de organisaasje ta.
Ja. Hâlde jo fan fakânsje?

Ja, hearlik. En ik hoegde net, ik hoegde net nei Spanje ofsa, nee, fierstente hyt. Mar ik fûn it wol moai om nei de bergen ta te gean.

Ja. En eilannen fûn ik ek prachtich, fyn ik noch steeds moai.
Aktive fakânsjes.

Want ik wie altyd beuzich.

En as jo jo yntinke dat jo moarn op fakânsje gean soenen, nei in bestimming nei eigen kar, watfoar gefoel soe dat jaan?
No dat fljocht it my no oan, want dan tink ik, want dan, dan moat ik in hiel soad regelje. Op de iene of oare manier krij ik dat dan net foar mekoar. Dus ik wit net mear wêr't ik begjinne moat.

En uh, no net mear. En dat ik tink fan oh, mar wêr kom ik dan terjochte? Wat as ik dêr ek wer sa'n panykoanfal krij?
Ja. Ja, dat snap ik.
Dus it frije is der gewoan fanôf omdat dit ynmiddels sa'n ding is.

Nee. En ha jo in rydbewiis? Dogge jo?

Ha jo ek in auto? Binne jo wat mobyl?

Oké. Ja. Dy pakke jo net gau mear om der even út?

Dêr bin ik wol mei stoppe, ja. Mar ik soe dy frijheid graach wer werom ha wolle.
Dan is dat ek in moai doel. Uh. Hoe uh, hoe ha jo, uh, hoe binne jo de lêste kear út de burn-out rekke eins? Wat hat jo doe holpen?
Uh, ja, toen, mar toen soe ik wer reyntegrearje, mar dat gie toen ek net, no, ik tink dat dat te betiid wie. Uh, ja, toen, mar toen soe ik wer reyntegrearje, mar dat gie toen ek net, no, ik tink dat dat te betiid wie. Uh, ja, ik hie in tydlik kontrakt dus ja, toen dêrnei is it allegear wat stilstean bleaun en toen uh, mar yn it begjin, toen, ja, hie ik wol it idee dat dat my holp. Uh, en ek, mar toen hie ik noch net dy panykoanfallen.

Hè, dus dat is.
Dat is eat fan de lêste tiid?
Ja, dat is eigentlik wat fan it lêste healjier, hè, earst wie it in kear en no ja, in pear maand niks en no, ja, no doar ik gewoan de doar net mear út. Dat is, ik tink, nee, dit is net, dit is net goed.
Heftich.

En hoe is jo finansjele situaasje?
No, ik ha it gelok dat ik wol wat sparjild ha, mar ja, sa helje ik myn pensjoen net sis mar.

Der moat wol wat, en ik mei ek wol werke, ik wol ek wol in bytsje nuttich wêze.
En krije jo in útkearing?
Ja, ik krij in útkearing.
Oké. Uh, fiele jo ek stress as jo neitinke oer jo finansjele situaasje? Of net sa bot?
No, ik probearje der net al te folle oan te tinken. Mar, nee, op 'e koarte termyn net, op 'e lange termyn tink ik fan ja, dan moat der wol wat, dan moat der wol wat gebeure.

Mar dat jout my noch de minste stress.
Uh. Ja. Uh, hokker stappen soenen jo sels graach ûndernimme wolle?
Uh. Ik wol sels gewoan in soad dingen graach dwaan. Ik wol ek wol graach nei bûten ta, mar ik wol hiel graach it, de eangst foar dy panykoanfallen is sa, is sa grut. Dus as ea ien my toch fertrouwen jaan kin hoe't ik dêrmei omgean moat, of wat ik, wat handich is.
Ja.

En ik fyn de besoarger hiel leuk.

Ja, ja. Dat soe ik hiel graach. En ik soe ek hiel graach wolle dat it my lukt om wer yn 'e auto te stappen en nei in freondin ta te gean. Dat ik toch sjen kin, no, dat ik myn sosjale kontakten wer wat werom, weromgean kin.
Ja.
Ja, dat uh.

No, ik hoopje echt dat ik se wer oppakke kin.

Ja, it hâldt my, it hâldt my wol tsjin.

En mei name dat ik bang bin foar de teloarstelling, dat ik, dat de oare seit fan nee, ik ha gjin tiid.

Tinke jo dat se jo begripe soenen? Jo situaasje?
Uh, ik fyn it lêstich om se it dúdlik te meitsjen, sjoch, as je siik binne, uh, toch even it foarbyld fan kanker, as je in keale holle ha, dan.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

Ja. Mar jo ha dizze ûnsichtbere sykte.
Ja. Myn omgeving sjocht it net.
Nee, dat begryp ik. Uh, fine jo it noflik om hannelingen yn in fêste folchoarder uh, út te fieren? Helpt dat ek yn, yn it minder ûnderfinen fan eangst?
Uh. Ja, ik bin fan mysels wol wat gaoatysk, dus as ik ergens oan fêsthâlde kin, oan in stappeplantsje, dan wit ik wol, dan jout my dat wol rêst.

En as we no ris neitinke oer jo deistich bestean yndiele neffens in fêst stappeplan, uh, dus gewoan jo normale dei, hoe soe dat derút sjen?
No, ik, it soe my, wat ik wol dwaan soe kinne is dat ik toch gewoan elke dei opstap, uh, opstean.
Ja. Earst fan bêd komme.
Earst fan bêd komme. En dan, no ja, dan wit ik net sa goed wat ik soms, soms dwaan moat. Mar as ik yts fan in konkrete opdracht yn 'e hûs dwaan soe kinne, dan is dat wol yts wat ik, wêrfan ik tink fan ja, dat kin ik wol dwaan.

Om healwei njoggenen bygelyks, of njoggen oere. Net te let, mar ek net te betiid. Uh, jo besykje dan binnen in healoere fan bêd te kommen. Uh, slagget dat net, is dat earst ek noch gjin probleem, dus dêr moatte je je dan net skuldich oer fiele. Mar dan kinne je yn alle gefallen al in soart wekkerwurdritme ûntwikkelje, dat je dan wekker wurde.

No, dan begjinne we dan mei brochje, jo ite Brinta, seine je. Drinke je ek kofje en, kofje? Of?
Nee, ik hâld net fan kofje. Mar in bakje tee, dat, ja.
No, dan begjinne jo de dei mei in bakje tee en in bak Brinta.
Gimbertee fyn ik altyd wol lekker.

Nee, nee. Nee, rooibos hâld ik net fan.
Nee. Uh, en dan kinne jo begjinne bygelyks mei in puzeltsje te meitsjen. De lytse dinkjes dêr't jo wat gelokkich fan wurde.

Uh, en dan sjen fan oké, wat kin der hjoed gebeure yn 'e hûs dat ik net slim fyn om te dwaan? Bygelyks túnkje as it moai waar is, as it wat minder moai waar is, kinne jo ek sizze, dan gean ik bôlebakken dus. Uh, no, as jo net te grutte bôlen bakke, dan kinne jo dat wol twa kear yn 'e wike dwaan, dan ha jo in moaie aktiviteit.

En op dy wize kinne je eigentlik al in soart fan fêst patroan of ritme yn jo, ja, yn jo deistich wêzen oanbringe. Ik tink dat dat al in moaie earste stap wêze soe, dan hoege jo noch net nei bûten ta, dus dan binnen je eigen feilige omjouwing. En dan kinne we, as wy oer twa wiken wer ôfprate, kinne we dan sizze, oké, gean we dan sjen oft we ien kear yn 'e wike in oere te kuierjen kinne.

Uh, ik tink dat dat wol moaie earste stappen wêze soenen. Of net?
Ja, dat, uh, dat liket my ek wol.
Wol noflik?

Nee. Want jo seinen, ik bin bang dat ik te lytse stappen set en dêrtroch eins de foarútgong net sjoch. Binne dit te lytse stappen yn jo holle? Of?
Wit ik, wit ik hiel earlik sein net.
Nee.
Oan de iene kant griist it my ek altyd wol wat oan en oan de oare kant wit ik fan, ik moat der, ik moat der no mei oan 'e slach.
Dat, ja, dat snap ik.

Ik tink dat dat wol ferstannich is. Uh, op basis fan dat jo hjir al in aardich tiidsje mei omtoffelje. En dat jo oanjouwe der sels net mear út komme te kinnen en dat it de lêste kear dochs wol fertuten dien hat. No is dit wer in oare situaasje as in burn-out fansels, mar ik tink dochs wol dat it miskien de drompel leger meitsje kin om de earste stappen nei bûten ta te setten. En it hoecht fuort net grutte, it hoecht net fuort in grutte hoemannichte pillen te wêzen dy't ik jo foarskriuw, mar uh, it soe grif wol helpe kinne.

Dêr bin ik wol fan oertsjûge. Ik tink, uh, as we dat besykje mei antydepressiva, uh, en mei it oanbringen fan in ritme, dan hoege we fuort earst net oer op slieppillen. Ek omdat jo oanjouwe dat jo wol dêr gau ôfhinklik fan, fan wurde. Uh, je soene wol bygelyks yn 'e earste pear wiken ek melatonine nimme kinne.

Uh, en dat kin gjin kwea as jo dêr in pear fan nimme.

Dat soe wol, ja, dat soe wol in goeie wêze, tink ik. Uh.
En dan ha ik miskien ek wer in bytsje mear fertrouwen dat it sliepen ek goed giet.
Ja. No haw ik de fraach noch net steld, fiele jo, dat is in frij heftige fraach, as jo der leaver net oer prate wolle, dan hoecht dat ek net. Uh, fiele jo jo suïsidaal?
Nee. Nee, ik wol mysels net tekoart dwaan. Ik ha wol echt dagen dat ik tink fan no, it is, hè, wêrom soe ik leve? Mar de stap om mysels echt dat oan te dwaan, nee, dy, uh, dy is net oanwêzich. Ik ha wol, wannear't ik tink dat dit myn leven is, dan wurdt it wol, wol hiel swart om my hinne.

Dêr wurdt ik wol hiel verdrietig fan. Mar ik ha tagelyk, ik wol, ik wol, ik wol sa graach oars.

Jo wolle wol.
Ik wol hiel graach dat ik wer sis mar fan foar myn achtentweintichste, dat ik dêrhinne kin.

Dus it is, uh, it griist my allegear oan, it is soms erch swart om my hinne en as dit it is, wat it is, dan, no, sakket my de moed wol hiel erch yn 'e skuon. Mar ik tink der net oernei om dan yts te dwaan.

Uh, stean jo josels ta om flaters te meitsjen?
Sommige gebieten wol en sommige gebieten net.
Hokker wol? Hokker net?
It is, uh, ik tink dat dat ek te meitsjen hat mei de ferwachtingen fanút sis mar âlders, hè, de onopgeleide lijnen en regels, hè, de ferwachtingen fanút thús. Dat dat uh, ik wol it wol graach goed dwaan.

Ja. Ik soe ek sizze, dat fyn ik ek ien fan de moaie earste stappen, uh, keapje in boekje, kin ek gewoan besoarge wurde, hoege jo net nei de winkel.

Ja, ik seach jo al wyt fuortlûken, ik tink, falt ta hear. Uh, keapje in boekje en it sil grif foarkomme dat jo wer in kear in flater meitsje en as dat bart, skriuw dan op, hoe fiel ik my hjirby? Uh, hoe grut is de flater? En wat is it gefolch derfan? Wat giet der no eins no mis? Hoe slim is it eins?

Uh, en op basis dêrfan kinne jo faaks josels uh, ja, it relativearje en wat oanleare dat it wol tafalt as je in kear in flater meitsje. No is de iene de oare net, mar.
Dat je it wat mear rasjonalisearje en
Ja, en jo kinne der wat bewuster fan wurde. En ik tink dat bewustwêzen ek in moaie earste slach is.

Uh, ik haw foar no in X oantal doelen opskreaun dêr't we it oer hân hawwe. Dat is op lange termyn, it binne allegear langetermyndoelen. Uh, jo wolle graach in partner fine.

En eventueel bern yn 'e takomst, as it jo, as it jo jûn is. Uh, jo soenen graach wer de âlde ik wurde wolle. Jo soenen gjin lêst mear hawwe wolle fan oanfallen en it draven wer oppakke wolle. En as lêste, wer in kear op fakânsje. No, dat binne fiif hiele moaie konkrete doelen tink ik, dêr't we nei ta wurkje kinne op 'e lange termyn. Uh, en ik tink dat it moai is dat jo dy ek yn 'e holle hâlde want dan witte je ek wêr't je it foar dogge, as it ûnderweis in bytsje dreech wurdt.

Uh, en dan soe ik sizze, dan prate wy oer twa wiken wer ôf. Dan begjinne jo mei de stappen dy't we no besprutsen hawwe.

Jawol, ja. En de, en de medikaasje? Dy?

Dat tocht ik.

Goed, dan hâlde we it foar no earst sa. Hawwe jo noch fragen oan my?
Nee, dat uh, no, de stappen. Want it, ik kin it wol as ik thús bin, dan kin it wêze dat ik net mear alles wit.
Ik set se wol op 'e mail foar je, dan ha je se altyd thús en dan uh, dan ja, dan ha jo dat ek gewoan swart op wyt en dan is dat maklik te ûnthâlden tink ik.
Ja, dat soe, ja, dat soe ik wol noflik fine.
Goed. No, dan dogge we it earst sa. Dan sis ik, oant oer twa wiken.
Oant oer, uh, ja, oer twa wiken.